Oké, no, wolkom.

Ik, ik bin hjir de húsarts.

Ik uh, bin fan 'e middei te tennisjen west. En eigentlik tidens it tennisjen, no, hie ik op in gegeven momint it idee asof der yts hiel fûl tsjin myn foet oan kaam. Mar ik seach eigentlik niks, ik tocht, miskien is it myn eigen foet west. Mar no, dêr hearde ik ek, tocht ik sels, in knappend gelûd. En myn linkerkût, dy docht no ek, no, behoarlik sear.

Frij stekkende pine.

Uh, no ja, ik tink dat dêr echt wol even yts misgien is.

Kin der muoilik op rinne. Uh, ja, nee, ik frege my eigentlik ôf wat der oan 'e hân is, want ik tennisje trije kear yn 'e wike en ik ha noch noait uh, ik ha wolris kramp hân of ek wolris in ferstûkte spier, mar dit is echt wol even wat oars.
Ja. En hast uh, in oar soart beweging makke as oars? Moast yniens snel útwike, of fanút stilstean bewege?
No, ik feroare wol fan rjochting inderdaad, op dat momint. Uh, mar ja, dat doch ik ek wol faker, dus. Ik hie net it idee dat ik yts hiel raars oan it dwaan wie, nee.

Ja, ja. En uh, dus do hiest wol it gefoel dat dyn, datst dyn spieren opwaarme?
Ja, nei myn idee ha ik dêr myn bêst wol foar dien.

Uh, en do seist, ik fielde in tik, fieldest ek dat der yts knapte?

It hearde wol asof der yts knapte. Dat fielde ik yn earste ynstânsje net metien, mar dêrnei fielde ik wol pine, dat ik tocht miskien is der wol wat knapt. Dêr bin ik eigentlik wol bang foar op it momint.

Uh, nee, ik ha earst noch even op it bankje sitten, even rêstich oan dien. En dêrnei hie ik ek frij gau troch dat er dus dik waard en dat ik der lêstich op rinne koe.

Dus toen bin ik eigentlik dizze kant op kaam.

Sûnder te kuoljen, dat ha ik fierder net.

Ik sil it even besykje. Nee, dat docht echt hiel sear.
Nee, ik sjoch it. Dat docht sear.

Ja, no ik moat eigentlik even dyn kût even besjen. Dus dan meist de broek wol even útdwaan en uh, hjir op 'e ûndersyksbank stean gean. Of lizzen gean, sitten gean. En dan moatst dyn foet omheech dwaan en ik besjoch him earst even om te sjen fan no, is er no folle dikker as de oare? Ja, ik sjoch inderdaad, hy is folle dikker as de oare kant.

Ja, sjoch, faak dan binne der ek wat bloedfatsjes dy't dan wat, wat in opdonder krije, dus dêr krijst in blau plak fan. Dat kin gjin kwea hear.
Nee, no, it blau plak, dêr hie ik my ek noch net sa drok om makke inderdaad.
Nee, net dwaan. Nee, mear, de pine is it mear tink ik.
Ja, presys. En it gelûd dat derby siet.
Ik wol, ik pak even dyn foet beet en ik fiel even oan de ûnderkant by de kût en dat doch ik ek even by de oare kant. En dan ja, docht dat sear?
Ja. Nee, nee, dat docht links wol, dat fernim ik wol inderdaad.

Ja. Ja, ja. Ja, ik doch foar de sekerheid dyn temperatuer noch even. Hast oare klachten fierder?
Nee, ja, der binne wol, neidat it gebeurd is, dat ik ek wol in bytsje mislik wie.
Ja, ja.
Mar fierder net in soad, nee.
Nee, nee, it is echt.

Fan de pine kinne je natuerlik ek mislik wurde. No, ik ha it even besjoen en ik tink datsto in swypslach hast yn 'e kût.
Oké.
En dat uh, dat betekent dat der in, ja, toch troch in ûnferwachtse beweging, en ja, wêr dat presys troch komt, dat is net altiten dúdlik. En kin dêrom ien it wol krije, de oare net, ek al binne je hiel sportyf, it kin gebeure. Mar dat betekent dus dat der in skuorke yn 'e kûtspier sit.
Oké, dus do seist skuorke, mar dat, no it fielde hast asof der yts helemaal ôfskuord is, mar dat is dus net dwerstroch.
Nee, nee. It kin wol hiel pynlik wêze, uh, mar op sich, as dit it is, dan ja, hat it eigentlik mei rêst en foarsichtich wer bewege, moat it wer oergean.

Nee, dat is eigentlik net nedich. It is wol sa, asto, as it net opknapt, hè, want dat kin nei in wike mar dat kin ek wol echt wol seis wike duorje foardat it oer is. Mar as der helemaal gjin ferbettering is, dan is it wol ferstannich datst oer, datst nije wike of dy wike dêrop even kontakt mei ús opnimst. Asto, dyn foet yniens ek wer folle dikker wurdt, en do krijst der oare pine oan, of hy wurdt glânzjend, wurdt read. Dan moatst ek belje, want sjoch, wierskynlik kinst wat minder bewege, hè, dus it advys is ek om him omheech te hâlden. Jo moatte foarkomme dat jo tromboaze, hè, in bloedpropke yn 'e, yn 'e faten ûntwikkelje.

Dus do moatst it wol yn 'e gaten hâlde.
En dy swolling, dy soe dus ôfnimme moatte no eigentlik.
Ja, hâld him omheech.

Kinst him noch in pear dagen yts fan tweintich minuten even kuolje, op de swolling. En fan de klachten kinst ek foarsichtich rinne, soe ik no hjoed of moarn noch even net dwaan, mar dêrnei wol probearje. Lytse bytsjes en steeds in bytsje mear opbouwe.
Oké. Dus no, lytse bytsjes, dat betsjut tink ik gjin tennis de kommende wiken?
Nee, gjin tennis de kommende wiken, nee.
Hast dêr ek in idee fan, hoe lang oft dat dan duorje kinne soe?
Ja, dat, dat leit deroan. Asto bijvoorbeeld oer twa, trije wike helemaal pinefrij bist, meisto wer tennisje. Mar asto nei twa, trije wike tinkst fan ik kin rinne, mar as ik te lang rin net tennisje, want dan hast, hè, wat stilstien.

Dus even oanfiele en even rêstich oan.
Ja, en dat is by de iene en de oare, dat skeelt nochal wat, hè. Dus it is noait al helemaal te sizzen, uh, ja, hoe snel oft dat giet.
Tsjek. En de, is dit ek yts wêr't ik oanlis foar ha kin? Kin dit my rjochts dan ek oerkomme, of is it, no, do seidest, it komt troch de ûnferwachte beweging, mar.
Ja, en soms komt it ek yniens yn stilstean. Hear ik ek wolris fan minsken, dat dat wol gebeurt.
Oh, no, klinkt ek gesellich.
Uh, ja. En sjoch, it advys is echt wol, ast beweechst, waarmje dyn spieren goed op. Mar wêr't it presys troch komt, ja, it is ek wol in bytsje pech wat je soms hawwe. Even hè, of bijvoorbeeld as je boven de fjirtich binne, no, gebeurt dat sneller. Mar it foarkommen, ja, dat is echt wol de opwaarming, ja.
Opwaarmje is dus wol hiel wichtich, ja.
No, as je hiel vermoeid binne en net fit binne en je gean dan bijvoorbeeld noch hiel yntinsyf sporten, is de kâns ek grutter dat sokyts gebeurt.
Oké. No, dan hie ik noch ien fraach. Do hiest it no oer, no, in protte rêst nimme, binne der ek noch oare opsjes? Datst seist fan ja, mar we kinne, wit ik it, in operaasje dwaan om dat herstel te fersnellen? Of uh?
Nee, nee, dan bist eigentlik langer ûnderweis, ja. Ja, en dan meitsje se it iepen. En sa'n spier hat inderdaad wol in opdonder hân, mar dy groeit wer fêst. En ast wol in operaasje dochst, no ja, dan makkest eigentlik allinnich mar mear skea.
Ja, want bijvoorbeeld, nei it revalidearjen dan, ha ik dan oan dizze linkerfoet ek in gruttere kâns dat it wer gebeurt? Of dat ek net?
Dat durf ik dy net te sizzen, nee. Nee, wit ik net, nee. Ik ken pasjinten, dy hawwe it hân en noait wer hân en in oar dy hat it wol wer ris hân, ja. Ja.
Oké. No ja, ik fyn it wol spannend.

It is even ôfwachtsjen dan, tink ik. Ja.
Ja, it is ôfwachtsjen. Nogmaals, as it net opknapt, even oan 'e bel lûke. En asto, dat dy foet inderdaad of dy kût dikker wurdt, dy begjint te glânzjen, de pine wurdt oars, wol even oan de bel trekke, want dan, dan wol ik dy graach weromsjen.

Ja, dus it rinnen, dat, sadree't myn foet dat oankin, dan kin ik dat wol wer dwaan.
Ja, en dan ek net gelyk kilometers rinne, mar echt, echt

Sterkte.